Goeiemoarn.
Ja, ik bin hjir, want ja, ik ha lêst fan echt bûnzjende pineholle. Ik ha it, ja, de lêste twa jier hân. Jier hân, fanôf de lêste trijemoannen wat heftiger. uh. Uh, ja, en wannear't ik echt in, ja, oanfal ha, dan kin ik echt de hiele dei eigentlik niks. Uh, ja, ik ha dan echt lêst fan sis mar, ja, echt ljocht en gelûd en dus ik moat eigentlik gewoan thús wêze yn in donkere keamer en ja, eigentlik gewoan lizze en sliepe en dat is it. Uh, ja, en ik bin hjir ek hjoed, omdat ik merk, ja, ik kin net echt goed mear funksjonearje yn myn deistich libben eigentlik, want ik krij, ja, der konsintraasjeproblemen fan en dat ik net nei in skerm sjen kin dus no bin ik net echt, ja, goed te berikken. Uh, ja, en der binne soms wol triggers dy't it wat heftiger meitsje, mar it is soms ek dat it echt fielt asof it út it niks komt. Uh, ja, en foaral it gebeurt ek faak as ik min sliep of dat ik, ja, op stap gean of dat wat alkohol hân ha. Uh.
It komt dus yn oanfallen, as ik it goed begryp?
Ja, it fielt soms, ik fiel it wol oankommen sis mar, dus dan, op dy mominten, dan wit ik dat ik even sitte moat of even fuortgean moat. Dus soms ha ik wol in bytsje in warning wannear't it gebeurt, mar soms fielt it ek echt asof it út it niks komt. Dat ik, ek as ik soargje dat ik, ja, gjin alkohol drink en goed sliep, dan soms krij ik it asnoch. En foaral de lêste pear moanne mear. Uh, en ik fiel my ek soms, net altyd, mar ek faker, ja, dat ik wat mislik fiel. Dat ha ik foaral tink ik as ik echt opstean op dy mominten of dat ik, ja, ik wit eigentlik net presys wat it is, mar ik, mar ja, dat is gewoan in ekstra ding derby, dat ik soms ha. Ja.
Dus it is pineholle mar fierders kinst eigentlik ek net mear goed funksjonearje, begryp ik wol.

Hast fierders gjin útfal? Fan datst seist fan, kwa praten, it wol minder, of uh, hè, ik ha útfal fan de earms of fuotten.
Uh, net dat ik wit. Oh ja, it is goed om te sizzen dat ik ek de pine allinnich oan de rjochterkant fan myn holle ha, of fiel, dus ik fiel it net oeral. Uh, ja. Ik wit net, ik merk soms dat ik echt dy oanfallen ha, dat ik net mear goed herinnerje kin wat der allegear gebeurd is, dus it kin miskien wêze dat ik wol dat gefoel ha yn myn lichem, mar.
Nee, it is net dat je sizze fan ik kom net mear út 'e wurden, ik ha in skeefsteande mûle.
Uh, nee.

Oké. No, dat is yn ieder gefal belangryk om even út te sluten.
Ja, inderdaad, yes.
Uh, dus it is faak oan de rjochterkant uh, it komt echt yn oanfallen. Uh, ha je wolris, komt der fierders ek wolris migrêne yn 'e famylje foar?
Uh, ja, neffens my wol. Myn tante hat faak lêst fan migrêne, migrênes.

Ja, en nimme je dan, as je sa'n oanfal ha, ek pynstilling?
Ja, ik nim wol parasetamol en ik doch myn bêst om dat wol mear, ja, wol faker te dwaan. Uh, mar ja, ik merk dat it net, it helpt wol, mar net genôch foar myn gefoel.
Oké. En as je sa'n oanfal ha, sjogge je dan ek in soart fan in aura?
Uh, ik tink it net. Uh, mar ja, ja, ik ha wol yn dy mominten dat ik echt gewoan sitte moat en gewoan myn eagen tichtdwaan moat en ja.

Ja, it bliuwt eigentlik hast altyd de hiele dei. It giet de hiele dei troch.
Ja. Mar net meardere dagen? It is echt ien dei en dan is it wer oer?
Uh, soms wurd ik wol wekker, dan ha ik migrêne, mar ja, normaal dat it meardere dagen trochgiet, tink ik net. Mar ja.
En sit der ek in patroan yn? Dat je sizze fan no ja, ik merk, ik ha it om 'e fjirtjin dagen? Of ik ha it bijvoorbeeld foaral yn de wykeinen?
Uh, ik tink net dat der echt in patroan is. Allinnich ik ha ek, sjoch, ik ha it gefoel dat it no wol wat mear faker gebeurt. Uh, ja, ik ha it wol op bepaalde mominten, der binne wol dingen sis mar, as ik min sliep, dan wit ik hast automatysk dat dat gebeuren giet, dus dan doch ik myn bêst om dat foar te kommen. Ik ha soms ek dat as ik in bytsje strest bin, dat ik ek der lêst fan krij, mar ik tink kwa patroan, kwa echt welke dagen it gebeurt of welke mominten, ik wit it net. Soms fielt it echt hiel random, echt út it niks.
Oké. It is al wol goed dat je witte fan wat triggert it, hè, dan kinne je dat yn ieder gefal oanpakke. Uh, kwa migrêne, ja, by frouwen kin dat ek hormonaal wêze, dus fandêr dat ik ek freegje fan hé, sit der ek in patroan yn, dat it om de fjirtjin dagen is of ien kear yn 'e fjouwer wike, dan, no ja, dan witte je fan dêr kin it mei te krijen ha. Uh, en it is inderdaad wol, bepaalde dingen lokke it faak wol wat út. Hè, dus faak inderdaad wat uh, te weinich sliep, stress, of as je sizze fan no ja, krije je alle dagen kofje en yn it wykein krije je gjin kofje, kin dan bijvoorbeeld, hè, de kafeïne dy't deryn sit kin it dus ek útlokke. Dus as dat bijvoorbeeld uh, hè, yts is dat je sizze fan ja, wykeins drink ik gjin kofje of thús drink ik it net en op it wurk wol, dan is dat wol in faktor wat it triggerje kin. Hè, sa binne der meardere dingen dy't it útlokje kinne, mar it is foar je inderdaad sels even in dagboekje meitsje fan no ja, wannear ha ik klachten en wat is dêroan foarôfgien, dat je foar jesels even goed útsykje kinne fan no ja, wat is de trigger hjiryn.

En dan echt dy trigger oanpakke.

En op it momint dat je klachten ha, kinne we eigentlik wol behannelje. Je sizze wol, parasetamol helpt my net hiel folle, uh.
En it helpt foaral ek net echt tsjin dy mislikheid. Ik merk, ik tink dat ik, ja, ik freegje my ôf, is der wol yts, wol medisinen beskikber tsjin, ja, gewoan de mislikheid? Eigentlik, miskien.
Ja, dat is der wol. Uh, mar der binne meardere mooglikheden kwa medikaasje tsjin de migrêne. Uh, en dêrby moatte we eigentlik even tegearre sjen fan wat is fan wijsheid. Want uh, dan is it, hè, want ik kin pillen jaan foar allinnich op it momint dat je in oanfal ha, uh, of we kinne eigentlik elke dei ien of twa pillen jaan sadat je gewoan minder oanfallen ha. Dus dêr moatte we eigentlik even tegearre nei sjen, fan wêr, ja, hoe faak ha je pineholle? Hè, fan is it wykliks of is it ien kear yn 'e maand. Dat is eigentlik foaral even goed om te witten. Fan en hoe fersteurt it je wurk ek en kin je noch gewoan, hè, goed je wurk dwaan en krije je noch genôch rêst en sliep. Uh, want dat is, ja, foaral even fan belang, hè, fan hoe faak gebeurt soks. Ha je behoefte om uh, allinnich by in oanfal te nimmen, of sizze je fan, no ja, dit gebeurt my te faak, ik wol toch yts mear dan dat?
Uh, ja, ik merk, ik tink dat ik wol, dat ik eigentlik in parasetamol nim wannear't ik wit dat ik, of wannear't it al gebeurd is. Of dat ik

Eigentlik, ja. Dus ik doch it net elke dei sis mar, dus miskien is dat wol yts dat ik ja, dwaan kin, dat we feroarje kinne.

Hè, want uh, as je sizze fan ik nim allinnich pillen by in oanfal, dan kinne we parasetamol, of as je sizze fan ja, dat is net foldoende, kinne we noch in sterkere pynstiller sa as ibuprofen of naproxen jaan, of in triptaan. Triptaan is echt tsjin de migrêne. Eventueel kinne we dan ek noch wat jaan tsjin de mislikheid. En de pynstiller dy't je dan krije, dy soarget derfoar dat de pine wat minder erch wurdt, hè, of dat it sneller fuortgiet. Uh, je moatte dan wol de pynstillers allinnich brûke op it momint dat je dus ek migrêne, hè, dy pineholle op fielen. Uh, it is net sa dat je dan minder faak in migrêne-oanfal krije. Dus it is echt it behanneljen fan de migrêne-oanfal sels. Hè, dus op it momint dat je pineholle krije, dan moatte je eigentlik binnen 30 minuten neidat it begjin fan de pineholle begjint sis mar, dan moatte je eigentlik, ja, dy pynstiller en eventueel wat medisinen tsjin de mislikheid nimme. Dan moatte je asnoch wol yn in rêstige en donkere romte wachtsje tot de pynstiller ek werkt en ja, as parasetamol bijvoorbeeld net afdoende is, kinne je der dan noch, hè, dy naproxen of dy triptaan by nimme. Uh, dus as it goed helpt, dan kinne je dat steeds ynnimme oan it begjin fan in migrêne-oanfal en dan inderdaad even de rêst pakke. Uh, mar op it momint dat je sizze fan ja, ik ha faker dan fyftjin dagen yn 'e maand, ja, je pynstillers nedich, dan kinne je eigentlik ek wer troch dy pynstillers wer pineholle krije.
Ah ja, oké.
Dus fandêr dat ik sis fan ja, hè, moatte we even sjen, hoe faak komt it no foar, hâld ek toch even foar jesels by fan wat lokket it út.

En op it momint dat je sizze fan no ja, dit komt te faak foar, dan kinne we dus sizze fan no, dan gean we mear ynsetten op in behanneling om oanfallen te foarkommen. En dat kin troch middel fan ja, in djoer wurd, in bêtablokker, of candesartan, dat binne ek middelen tsjin in ferlege bloeddruk, dus dan moat ik ek even de bloeddruk mjitte om te sjen fan no ja, hoe leech is dy, kinne je dat überhaupt ha, want as er al hiel leech is, dan kinne we dat der better net by ha.

Mar dat hâldt dan dus wol yn dat je elke dei in pil nimme moatte om dy oanfallen te foarkommen. Hoe't dat presys werkt, dêr binne we noch net hielendal achter. Uh, en je kinne likegoed dan noch wol migrêne-oanfallen krije. Mar it hat faak wol as foardiel dat as je in oanfal krije, dat je dan minder pynstillers hoege te slikken. Je ha wat minder kâns op bywurkingen troch de pynstillers en jo kinne wol gewoan trochgean mei de daaglikse dingen dy't je dogge, hè. Dus ja, je hoege minder faak siik te melden op it wurk. Uh, mar it is even sjen fan ja, wat werkt foar my. En ja, beide ha natuerlik wol de bywurkingen, dus we moatte al even sjen fan wat is handich, en mei name dy pillen dy't je alle dagen nimme, kinne je ek wer wat fermuoidheidsklachten fan krije. Je kinne dûzelich derfan wêze. Wêze, uh, it wat mislikheidsklachten ek jaan, hertkloppingen. Dus ja. it is net allegear sûnder bywurkingen, dus fandêr ek dat ik foaral eigentlik earst ynsette wol op allinnich pillen by in oanfal. Mar as je sizze fan uh, it komt toch noch te faak foar, ik moat eigentlik myn daaglikse dingen te faak derfoar dellizze, dan is der dus noch wol in mooglikheid om in standertpil te jaan, om te foarkommen, hè, dat dy migrêne-oanfallen komme.
Oké. Ja.
Stean je dêr ek achter?

Ja? Dan dogge we dat. Uh, op it momint dat je sizze fan ja, ik herken de migrêne net, dit is toch wol hiel oars. Of op it momint dat je sizze fan ja, ik krij problemen mei myn spraak of in ferminderde kracht yn earms of fuotten, belje dan ús dan gewoan fuort op 'e spoedlijn. Want dat binne wol tekenen, dat moatte je wol serieus nimme. En uh, dan skriuw ik earst even de parasetamol en in uh, ja, even ibuprofen en in triptaan foar, en ek noch even in middel tsjin de mislikheid. De apoteek leit jo fierders even út fan wat wêrfoar is. En dan moatte we, hâld gewoan ek even in dagboek by, fan wannear ha ik de klachten, wat ha ik naam, wat holp wol, wat holp net. En dan liket it my ferstannich as we oer fjouwer wiken nochris even wer in ôfspraak meitsje om te sjen hoe't it giet mei de klachten, oft it foldoende helpt. Uh, lês toch ek noch even thuisarts.nl nei om noch even ekstra ynformaasje nei te gean.

Uh, ja, ik hie, ja, ik wie benijd. Is dit, ja, tinksto dat yts is dat oait fuortgiet? Of is dit echt in, ja, groanysk ding? Of is dat te betiid om, ja, te beoardieljen?
Uh, dat is lêstich te sizzen. Ja, by de iene giet it wol oer, mar ja, it is mar krekt even fan wat is de oarsaak, hè, as it bijvoorbeeld in hormonale kwestje is, dan sjogge je faak ek wol neidat de oergong west hat, dat it allegear wat rêstiger wurdt. Uh, mar it is, ja, dat is even útsykjen ek fan wat lokket it út. En faak as je dy útlokjende faktoaren fuorthelje, dan kin it ek wêze dat je inderdaad, hè, it kin ek troch stress komme. As je de stress ferminderje, dan kin it ek wêze dat dy migrêne-oanfallen oergean. Dus it is, ja, lêstich oan te jaan en foaral ek even sjen fan wat lokket it út en kinne we dêr wat oan dwaan.
Absolút. En ik hie ien, ja, in lêste fraach. Wat kin ik it bêste dwaan op dy mominten dat ik echt in oanfal ha? Want ik bin der no wol oan, ja, wend, dus ik wit wol wat handich is, mar ik wie benijd, miskien hast wat tips of.
Ja, no, foaral wol direkt rêst pakke. Want dat is faak wat de minsken dogge, ik wol gewoan flink wêze en ik wol gewoan trochwerke, eigentlik werkt dat júst averechts, want dan wurde de klachten eigentlik allinnich mar erger. Dus it is belangryk om metien in pynstiller te nimmen. Je kinne it de kollega's ek útlizze fan hé, ik krij migrêne, ik moat nei hûs, of ik moat toch even, miskien kinne je dan mei dy pynstillers wol sizze fan ja, ik gean even yn in romte wêr't it donker is, dêr't ik even yn alle rêst sitte kin tot de pynstiller ynwerkt is. En ek, hè, kwa mislikheid, en dêr is oer it algemien wol in protte begryp foar. Want minsken dy't migrêne ha, dy sille dat ek wol snappe.

Om toch goed te lústerjen nei je lichem.
Ja, oké. Goed om te witten. Uh, ja, neffens my wie dat alles. Ik kin, ik ha, ik hie fierder gjin fragen, ik tink dat alles wol is.
No ja, lês it noch even nei op thuisarts.nl, want it is in protte ynformaasje om ynienen tot je te nimmen. Ik snap ek dat je net alles ûnthâlde kinne, mar ja, je kinne it ferhaal, hè, wat we no allegear besprutsen ha, kinne je ek thús altyd noch even neilêze yn je eigen dossier, hè, dat stiet online. Dan kinne je gewoan ynlogge mei je digid. uh, en de ôfspraken dy't we ek makke ha. En mochten je ek noch wol likegoed fragen ha, dan kinne je ek altyd toch noch even de fraach by my útsette fia it portaal fia it e-consult, dan kin ik dy altyd noch even wer beäntwurdzje. No, sille we dan noch even in ôfspraak meitsje foar oer fjouwer wike?
Ja. Klinkt as in goed plan.
No, dan dogge we dat. Uh, dat meie jo oars wol even fia de assistinte dwaan, want dan sil ik de folgjende pasjint oproppe. En dan set ik it der even yn foar de assistinte. Sjoch ik jo oer fjouwer wike wer.
Oké. En in noflike dei fierder.
Bedankt, ek sa.